Petear trije.
No, goeie.

Ja, dokter hat jo trochferwezen om mei my wat fierder yn kaart te bringen en dokter hat jo ferteld dat jo klachten, dat hy tinkt dat dy wat rjochting, wat we dan yn 'e folksmûle neame burn-outklachten, gean.

Dat freget my ek wol om wat troch te praten, om noch earst even te sjen, foardat we allegear stappen útsette, fan wat is der mear oan 'e hân. En ek noch even te besjen oft jo hjir yn 'e húsartsepraktyk goed op je plak binne, of dat we toch wat mear ûnder de klachten sit, dat it better is om nei in oar soart spesjalist te ferwizen.

Ja. En dat hie dokter sa ek ferteld, ja.
Ja, ûngefear wol, ja. Inderdaad. Ja, gewoan fierdere stappen fansels yn dit proses no.
Ja. Wat ik wol fijn fyn, want dokter skriuwt wol in pear dinkjes op en dy ha ik wol lêzen. Mar dat jo even jo klachten mei je eigen wurden fertelle, sadat ik fanút dat perspektyf ek wat in byld ha fan 'e klachten.
Uh, en dat giet dan oer dat ik min sliep, en dat it slieptekoart ek echt wol yn al myn daaglikse beuzichheden ynfloed hat. Uh, it is ek, ja, ik ha bijvoorbeeld lêst fan stimmingswikselings. Dus. En wat ik op it ynternet sjoen ha, liket it wol hiel fergelykber mei de symptoamen fan in burn-out. Uh, en dat giet dan oer dat ik min sliep, en dat it slieptekoart ek echt wol yn al myn daaglikse beuzichheden ynfloed hat. Uh, it is ek, ja, ik ha bijvoorbeeld lêst fan stimmingswikselings. Dus it iene momint kin ik dan alles wol oan, en op it oare momint bin ik dan ynienen hiel lilk of hiel fertrietlik en ja, dat merke je eigentlik kontinu. En dêr hat myn gesin dan ek bêst wol lêst fan. Want, ja, it feroaret echt in bytsje hoe't ik op situaasjes reagearje. Uh, normaal wie ik dêr bêst wol kalm yn, mar no merk ik dat ik gewoan, ja, in folle koarter lontsje ha en dat ik folle gauer reagearje en lêst ha fan bepaalde opmerkingen, et cetera. Uh, en foar de rest, ja, echt in tekoart oan enerzjy. It wurkjen slagget my sawat net en dan ek nochris kombinearje mei it gesinslibben, it is wat te folle fan it goede eins. Dat is it in bytsje koart tink ik.
Ja, no ja, op sich wol aardich helder. Uh, lit ik earst ris wat trochfreegje op sliepklachten. Hoe kenmerke dy sich? Falle je muoilik yn sliep, of falle je júst maklik yn sliep mar binne je ier en betiid wekker? Of ha je hiel folle hazzesliepkes yn 'e nacht? Hoe giet dat wat in bytsje?
Uh, foarnaamlik dat ik hiel lang deroer doch om yn sliep te fallen. Uh, en as ik dan einlik yn sliep fallen bin, dan ha ik nei myn idee noait echt in djippe sliep. Dan wurd ik gewoan faak wekker en duorret it dan wer hiel lang foardat ik yn sliep fal. En as ik dan úteinlik út bêd komme moat, dan wol dat fansels ek wer net. Dan is it miskien rjochting it ein fan 'e nacht foar myn gefoel toch noch slagge om sa'n djippe sliep yn te kommen, en dan moat ik der alwer út. Dus it is gewoan, ja, de nacht hat net genôch oeren nei myn idee om my fan myn djippe sliep te foarsjen.
Helder. En de wurgens, as je moarns út bêd komme, binne je dan earst fit en giet dan hiel hurd it oaljelampke leech, om it sa mar te sizzen? Of stean jo mei wurgens op? Hoe kenmerket sich dat troch de dei hinne?
Dochs wol mear dat ik opstean mei wurgens, ja. Dat echt wol gewoan de hiele dei troch, ja. Mar dat sil fêst net allinnich fysyk wêze, mar ek wol wat mentaal, dat ik gewoan gjin sin ha yn de dei, omdat ik wit dat ik wer de hiele dei wurch wêze sil en omdat ik wit dat ik wer al dy symptoamen hawwe sil. Dat alles wer hiel muoilik is, om it sa mar te sizzen. Dus dat ik dêrtroch net allinnich mei wurgens mar ek mei tsjinsin eigentlik út bêd kom.
En mei tsjinsin, is jo stimming de hiele dei dat alles wat tsjin stiet? Of dat je soms sels yn wurden as swiermoedigens de dei trochgean? Wat we tsjintwurdich dan ek faak wol depressyf neame?
Uh. Ja, dat fyn ik sels wol wer drekst in grut wurd dan om deroan te koppeljen.
Ja. Dat is in grut wurd.
Mar ik tink wol, ja, sjoch, der binne altyd wol mominten dat je it nei je sin hawwe en der binne altyd wol moaie dingen op in dei, mar gruttendiels, sjoch foaral de wurkdagen fansels en de mominten dat der in soad te dwaan is, dy binne gewoan swier, ja.
Ja. Hè, mar, it is net sa dat, want jo ha trije jonge bern, hoe âld binne jo bern?
Tsien, acht en seis.
Oh ja, de tropentijd des levens, om it mar op syn Hollânsk te sizzen. Ja, mar kinne jo noch wol wat genietsje fan de bern? As dy mei in ferhaal út skoalle komme, of?
Yn beperkte mate. Sjoch, fansels hâld ik enoarm fan se en fyn ik it altyd moai om te sjen as se leuke dingen dogge en de ûntwikkeling fan sa'n bern is hiel moai om te besjen, mar ik merk dat sy, no ja dat ha ik ek al mei myn partner besprutsen, sy hawwe gewoan dat sy soms in bytsje foar har gefoel op hun teannen om my hinne rinne moatte. Omdat ik sa lichtrekke bin, eins. En uh, dêrtroch, no dat fiel ik fansels oarsom ek wol wer, en dêrtroch genietsje we gewoan mei syn allen wat minder fan mekoars selskip. Dus ja, sy moatte foarsichtich dwaan mei my, en ik wol dat eigentlik net, dus ik bin hieltyd bewust mei dat ik my eigentlik net te folle gedrage moat as iemand mei in burn-out, by myn bern, want dan ha sy der wer lêst fan. Dus in soart fisieuze sirkel is it.
Ja. Hè, mar noch even dat stikje fan net genietsjen, hè, dat kenmerkt sich wol in bytsje sa as de húsarts en jo tinke dat dat yn 'e mol fan in burn-out heart, uh, ha je soms gedachten fan it hoecht allegear net mear foar my?
Nee, dat seker net. Ik snap de fraach, mar nee, ik sjoch altyd noch gewoan hoop foar de takomst. Dat is ek wêrom ik fansels no help sykje, ik wol gewoan dat ik wer moai alles op in rijtsje krij. Ik ha dat earder yn myn libben hân, ik wit dat it wer kin, ik wol gewoan dêr help by hawwe. Mar ik ha noch genôch om foar te libjen.
Nee, mar dat is altyd even belangryk. Jo begripe dat we dat as helpferlieners altyd even trochfreegje moatte, omdat, ja. En hoe trekt it syn wiksel op de relaasje mei je partner?
Uh, no, dy is wol hiel begrypfol west. Uh, dy, as yn, dy hat my ek meimakke doe't ik it earder dus hie, tidens myn stúdzje. Mar, no ja, it is wol hiel swier foar him. It is wol gewoan in soad. It is, de soarch foar de bern komt noch wat mear op him del. Uh, en, no ja, dat ik dan miskien úteinlik minder wurkje, is ek fansels finansjele druk der wer by. Dus ja, leuk is it net. Mar ja, hy is wol hiel begrypfol west.
Ja. No ja, dat lêste bringt my dan ek wol in bytsje, om ris te sjen, nei wat soe dit no útlokje? Hè, wat tinke jo sels? Ha jo dêr sels oannames by, of hat jo man wolris yts sein? Hè, ik hear no, ik moat hiel folle ballen yn 'e loft hâlde. Hè, trije jonge bern. Ik grapte al, de tropentijd des levens. Uh, en no ja, de financiën binne nedich. Binne der noch wat oare dingen wêrfan jo sizze fan hé, dat soe dat wolris wat útlokje kinne?
Uh. Kwa problemen dy't yn 'e takomst dan noch hjirtroch fersoarsake wurde kinne, sis mar?
No, op ien of oare manier hear ik jo sizzen fan goh, ik bin gûlerich, ik sliep min, ik kin de kop der net mear by hâlde. Wat soe dêr in oarsaak fan kinne wêze? Ha je dêr sels in idee by?
No, ik wit, omdat ik earder fansels ek wol in burn-out hân ha, wit ik dat ik dêr tink ik dus wol gefoelich foar bin. Uh, dat ik gau-achtich net omgean kin mei in hiele grutte lading wurk. Uh, en. Uh, en wêr dat weikomme kin. Ja, it is fansels in bepaalde mate fan perfeksjonisme dy't ik wol haw. Ik wol fansels graach alles goed dwaan, en op myn wurk sawol as yn myn gesinslibben en dan mei trije jonge bern en in drokke baan is dat fansels wol lêstich te kombinearjen. Kombinearjen. dus ja, foar myn gefoel is it wol foarnammentlik dat perfeksjonisme dat dan miskien dit triggere hat.

Ja, ja.
Want toen, ha je helpferliening hân, om dat ynsicht op te dwaan?
Ja, dat wie doe foarnammentlik gewoan universiteitshelpferliening. Ik hie doe ek net it jild om sis mar allegear psychologen en alles derby te heljen. En je hiene dan fansels fanút de universiteit wol it oanbod om in studintepsycholooch te nimmen. En dêr bin ik wol troch aardich wat sesjes hinne gien. Ik tink, yn totaal, bin ik dêr in jier mei dwaande west.

Uh, en foardat ik it wer in bytsje op in rijtsje hie. Doe hie ik sowieso ek al wat stúdzjefertraging oprûn en doe't dat ienkear sa wie, doe't dy konklúzje ienkear lutsen wie, wie it ek wol wer yts, joech dat wat mear rêst. Dat wie fansels net fijn foar myn perfeksjonisme, want dat is net helemaal goed gien, mar it wie sa, it koe net mear oars. De stúdzje koe ik net mear helje yn de tiid dy't derfoar stie, dan ha ik wat mear tiid, dan ha ik ek wer wat mear rêst oanbrocht. Dus dat wie doe tink ik wol de kombinaasje fan studintepsycholooch en oké, ik moat no toch stúdzje útstelle, no, dan ha ik de rêst ek wol wer om rêstiger al myn fakken en opdrachten en tentamens op te pakken.
En, hè, jo beskriuwe dat de latte altyd wat heech leit, dat je jesels wat ûnder druk sette. Sit dat noch wat mear yn je gestel, sis mar, binne dat de famyljegenen? Herkenne je dat by je mem of heit ek? Of hat dat wat mear te krijen mei allegear boadskippen dy't je krigen ha froeger? Hè, dus is it yts dat je jesels oplizze, of sizze je nee, mar dat ha ik echt meikrigen? Of binne dêr bepaalde omstannichheden west yn jo ferline, dy't dat útlokke ha?
No, ik tink net dat dat út myn famylje per se weikomt. Ik bin wol de âldste dochter, dus dat ha ik dan altyd wol, miskien, mysels in bepaalde standert meijûn. Standert meijûn en mysels soms wat fergelike fan oh ja, je moatte it wol gewoan goed dwaan want je binne de âldste dochter ofsa. Dat ha ik it idee. Mar ik tink dat it foaral weikomt út in bepaalde gewenning oan ergens goed yn wêze en dat dan trochsette. Dus dat ha ik dan altyd wol, miskien, mysels in bepaalde standert meijûn en mysels soms wat fergelike fan oh ja, je moatte it wol gewoan goed dwaan want je binne de âldste dochter ofsa. dat ha ik it idee. mar ik tink dat it foaral weikomt út in bepaalde gewenning oan ergens goed yn wêze en dat dan trochsette wolle. dus dat is dan dat fenomeen fan jonge minsken dy't op 'e basisskoalle hiel bot útblonken, doe op 'e middelbere skoalle blonk ik ek noch wol út, mar wiene der al mear minsken yn myn klasse dy't útblonken. dus wie dêr iemand mear gelyksteld en dan, op de middelbere skoalle is dat tink ik echt wol wat wurden fan oh ja, oké, ik kin net mear alles mei twa fingers yn 'e noas dwaan, sis mar. Ik moat wol gewoan myn bêst dwaan foar sommige dingen. En dan woe ik eigentlik noch hieltyd foar dyselde fakken deselde sifers helje, ûndanks dat ik miskien yn natuerkunde net like goed wie as dat ik altyd al west hie yn taal. Bijvoorbeeld.
En, want we dogge as minsken faak gedrach dat ús ek wat opleveret, hè. Even los fan dat we dan miskien sizze fan goh, wat in priiskaartsje it is en wat dat allegear klachten útlokt, mar wat soe it jo opleverje oan dat streefnivo? Wat is dêr fijn oan?

Fan as it wol slagge wie, sis mar?
No ja, wat driuwt je om dy latte sa heech? Is dat wurdearring fan oaren? Ja, no folje ik it yn, mar betink der sels ris wat by.
Ik tink, ja diels gewoan, dat je graach de standerten helje dy't je foar jesels sette. Uh, en no ja, oars dan fielt it miskien asof je jesels in bytsje teloarstelle. Ek al binne dy standerten te heech, dat is dan basearre op hoe't dat earder wol allegear slagge. En dan no, yn in oare situaasje, wurdt it allegear wat lêstiger. Uh, en ja, gewoan dat jesels net teloarstelle wollen. Ik tink net dat it by my per se sa bot te meitsjen hat mei it net teloarstelle wollen fan oare minsken. Minsken, want uh, no ja, ik ha oer it algemien net hiel bot dat ik de mieningen fan oare minsken my bot beynfloedzje. Is foaral tink ik mysels en gewoan dat ik mysels dan ek wol fergelykje mei oaren. Dat ik dan mear tink fan oh, mar sy kinne dit, wêrom kin ik dat dan net? Uh, echt sa'n ding dat ik dan altyd ha, is fan oh, mar ik bin sa âld en doe't dizze persoan sa âld wie, hat dy persoan dit en dit al dien, sis mar. En ja, miskien ek wol in lyts stikje oansjen ofsa. Ik fyn it wol leuk as ik yts goed doch en dat oare minsken sjogge dat ik yts goed doch. Uh, dus dat gedeelte wol, tink ik.
No, je ha al aardich wat sicht op fan hoe't de klachten wat yn elkoar stekke. We hiene no even in útstapke makke nei je studintetiid en wat toen holp. Mar dat wie omdat je de eksterne druk toen fermindere ha, hè. Mar dat wie omdat je de eksterne druk toen fermindere ha, hè, mar dat wie ek yts dat je sels dien ha. Mar ha je oer de situaasje no al tocht fan wat moat ik ris dwaan? Fan ik moat dit dwaan, dat dwaan? Of binne der suggestjes fan je partner west. Dy't seit dit of dat? en wêrfan je tinke nee, dat wol ik net. Of? ha jo sels oplossingen betocht?
Ja, sjoch, it leafst soe ik fansels alles trochdwaan sa as ik wend bin. Dus gewoan myn baan, even folle wurkje as dat ik foardat ik yn myn burn-out kaam, dat die. Even folle tiid bestede oan myn bern as dat ik dat die. Even folle tiid oan freonen, oan myn partner, et cetera. Mar dat tink ik dus net dat dat realistysk is op dit momint. No is dat miskien yts dat je úteinlik stadich wer opbouwe kinne, dus dêr ha ik wol hoop. Uh, mar oant dy tiid, foar it opbouwen, moatte je it earst ôfbouwe. Ja, ik tink dat ik mysels gewoan hiel bot de tiid gunne moat. uh, en foaral earst in tiid dus wêryn't ik, ja, gewoan minder eksterne druk dochs wer ha. Want dy eksterne druk dy't ik no ha, dy kin ik blykber net oan. En der is wol romte binnen myn baan en binnen ús finansjele situaasje om wat op te bouwen sis mar, uh, ôf te bouwen bedoel. Uh, dus om dêryn gewoan yts minder oeren per wike te wurkjen en dat úteinlik wer in bytsje op te bouwen, hoopje.

Even wat wiisheid fan de helpferliener tuskentroch, jo sizze eigentlik even yn in tuskensin, it is hiel belangryk dat je al sjoen hawwe nei fan wat binne de mooglikheden, dus miskien de wurkdruk wat ferminderje, toch wat minder oeren. Mar yn in tuskensintsje toch ek de hoop dat it dêrnei wer sa fierder gean kin sa as it wie.

En no wol ik net de bringer fan slecht nijs wêze, mar meastal moat der ek wol struktureel wat feroarje, omdat der yts is wat yn dit patroan útlokjend wêze kin. Dat is net altyd sa, mar seker as minsken wat beskriuwe fan it aard fan it bistje is dat ik toch de latte yn mysels, en dan sitte we mei oerbelêstingsproblematyk, of miskien dat hiele, wat swiere wurd, uh, burn-out. As dat wat út je bestel komt, dan moatte je toch struktureel dêr wat mear oan dwaan. Hè, en is it tafallich in bepaald projekt dat yn in útsûnderlike omstannichheid, en jo ha net op jongere leeftiid ek al wat kwetsberheid sjen litten, dan kin it soms inderdaad soms puer dêr de oplossing. No, gean we even. Mei ik dat sa tuskentroch even sizze?

Dat is belangryk, omdat minsken mei dit soart klachten eigentlik altyd. No, dan doch ik even, fertel my welke klusjes ik moat dwaan en ik gean wol even wat minder wurkje en dan.
Kin it der allegear wol wer by.
We delen een pas en alles was weer zoals het was. Om it sa mar even sein te hawwen. Mar sa giet it net. No werom. Wat minder oeren wurkje. Dat soe wat opleverje kinne. Litte we dêr nochris wat fierder nei sjen. Op welke levensgebieten soe der noch wat mear gebeure kinne?
Uh, no ja, sa as ik al wol beskreau, is de ôfrûne tiid, wêryn't ik dus net sa lekker gie, is it wol lêstiger west foar myn gesin. Uh, dus dat wol ik dan wol mear prioriteit jaan. Uh, dus ja, ik wol wol myn bern eigentlik wer foarby hun gefoel fan oh we moatte even foarsichtich mei mem dwaan. Dêr wol ik se wol wer foarby helpe eins. Ik wol wer lekker wat mear dingen mei hun dwaan, en wer in bytsje dy âlde, gesinsbalâns weromfine.
Oké. Dan ha we de kapstok, hè, it heakje ha we. Dat is graach watst wolst. As ik no ris ferburgen kamera's yn dyn hûs hingjen hie. Dat is net echt sa, hear. Mar hoe soe ik dat dan sjen? Wat sjoch ik dan? Wat docht mem, wat seit mem? Of?
Ja, gewoan, as yn, ik fyn it lêstich om yn te skatten wat presys no myn bern foar harsels hâlde, wat se normaal mei my diele soenen. Of wat se net oan my freegje, mar wat se normaal wol oan my frege ha, dat wit ik net. Ik net, omdat, no ja, omdat sy dat dus foar harsels hâlde, yn elk gefal. Mar ik wit wol, ik merk it yn hun gedrach en ik hear it ek op sich wol yn bepaalde ûnderdielen fan myn partner. Uh, en yn dy sin is it foarnaamste ferskil dan wannear't it goed giet, is dat sy gewoan my alles fertelle wat sy my normaal ek fertelle soenen, en alles fan my freegjen doarre wat se normaal ek fan my freegjen doarre. Dêr ha ik gewoan net de enerzjy foar. En dêr hoopje ik wol dan wer wat romte foar yn te bouwen.

Hè, mar dêr moatte wat stapkes ûnder. Mar ik lit it even, want oars dan wurdt it sa'n eksamen, yn plak fan, hè, mar litte we dit even nimme. It wurk ding is wat konkreter, hè, kinst by de sjef freegje, mei dyn partner oerlizze, fan goh, wat minder oeren en hoe kinne we dat finansjeel dwaan. Dat is al wat konkreet. En mei de bern soene we sjen moatte nei wat in lytser stapke.

Ik parkearje dat earst even, omdat ik earst even sjen wol. Want mem moat earst wer wat enerzjy krije en mem moat net de neiging ha tot prikkelberheid. Dus wat dochsto oan lichaamlike beweging en oan ûntspannende dingen foar dysels?
Uh, lichaamlike beweging. No ja, ik fyts wol gewoan altyd nei myn wurk en dêryn krij ik wol myn sis mar deilikse beweging nei myn idee. Uh. As ik dêr sis mar tiid foar ha, dan draaf ik graach wol hurd. mar no ja, de tiid, dy is der wat minder. En foardat ik begûn mei wurkjen sylde ik ek altyd wol in soad. Soad, mar no ja, ek dêrfoar is no gewoan minder tiid. dat wie sowieso foardat ik ek in burn-out hie, wie dat al wat lêstiger te kombinearjen mei in njoggen oant fiif baan en bern derby. Dus dan waard it silen wat beperkt ta in deike mei wat freonen op it wetter sa no en dan.

No, yn 'e simmer en yn it foarjier, yn 'e waarme tiden wat faker, dus dan it leafst ien, twa kear per moanne, tink ik dan wol. Yn wykeinen fansels.
En dat hurddraven, hoe faak diest dat?
Ien kear per wike ûngefear. Ja, dat woe ik it leafst dan altyd foar it wurk dwaan en dat wie dan faak op de dei dat ik net wurke. Mar dat ek, no ja, op dy dei dat ik dan net wurke, hie ik dêr ek gjin enerzjy mear foar oer dan de ôfrûne tiid.
Nee. Want burn-out klachten is dan, as it ware, datst de spanningen steeds ophâldst foar dysels, hè. Sjochst nei hiele lytse dingen, uh, want nimsto op dyn wurk wat pauzes? Of wurkest hurd troch? Of hoe giet dat?
Nee, ik bin ek wol hiel bot fan dat sosjale kontakt mei kollega's. Dus ik fyn it ek wol belangryk om yn myn pauze gewoan even mei syn allen even te sitten en even net mei wurk dwaande te wêzen.
Oh, oké. Dêr nimst wol tiid foar, oké, dat is moai.
Ja, it is mear tink ik gewoan, ja, de kombinaasje fan al dat wurk wol en dan binnen kantoar, hâld ik my dan wol gewoan oan myn oeren. Mar as ik merk fan oh hé, ik kin hjir noch wat ekstra foar dwaan of hjir noch wat ekstra foar dwaan, dan gean ik wol gau-achtich op in jûns ek noch even in mail bywurkje en noch even, toch even in ekstra blik op dit dokumint werpe, et cetera.
Oké.
Dus ja, dêryn, as yn ik doch wol mear as dat ik dwaan moatte of kinne soe, sis mar binnen myn kontrakt. Uh, mar ik fyn op kantoar dan dy sosjale bining wol belangryk.
Dus dêr nimst wol sa no en dan even in stapke werom, dat even de hersenen wat rêst krije kinne. En watfoar fêst patroan hat dat jûns noch even op 'e mail of dat soart dingen sjen? Is dat iedere jûn of is dat ien jûn yn 'e wike?
Dat begûn mei ien jûn yn 'e wike en dat waard hieltyd mear, want ja, dat waard doe gewoan in bytsje yn myn holle normaal, sis mar. Dat ik gewoan tocht fan no ja, no oké, noch even sjen op 'e mail en dan kaam dêr noch wer in aksjepuntsje wei en koe ik noch even dêrnei sjen en oh, ik ha moarn dizze fergadering. En, no, as ik dit en dit en dit noch doch, bin ik dan better foarbereid as dat ik oars wêze soe, en dat begûn rêstich en dat waard hieltyd mear eltse jûn eins.
En wat soe der gebeure ast dat wer wat minder dochst, of miskien wol helemaal net?
Uh, no, it is wat lêstich omdat ik jûns faak yn myn ientsje noch wekker bin. Myn partner giet wol aardich betiid op bêd faak en ik bin dêr noait hiel bot fan west. Uh, no ja, helemaal no't ik wit dat it my net mear slagge om op 'e tiid yn sliep te fallen, merk ik dat ik dan tink, no dan bliuw ik mar langer wekker. Dus gean ik dan achter myn laptop sitten. En dan is der gjin kontrolearjende faktor, sis mar. Uh, dus ja, ik ha ek wolris, as yn, dan neitocht fan miskien moat ik mar gewoan myn partner freegje om al myn laptops yn te nimmen ofsa, as hy op bêd giet. Sokssawat. Want sels kin ik dêr dan muoilik ôfbliuwe sis mar, dat is toch echt, dêr ha ik net de dissipline foar sis mar, om dan te sizzen oké, nee, ik reitsje myn laptop net oan, ik gean der net mei dwaande. Dat is toch te ferliedlik sis mar.
Ik sjoch je wat laitsjen by it wat frjemde idee fan dan moat ik as in lyts bern myn spul mar ynleverje, mar soms helpe hiele frjemde ideeën.

Soe dat wat kinne wêze dat miskien jo him dêryn net belûke, mar it spul jûns op 'e sliepkeamer delsette as hy op bêd giet?
Ja, ik tink dus dat it wol helpe soe. Mar it fielt gewoan dat ik dan op dy manier dêrfan ôfhinklik bin, dat ik net gewoan sels dat oan 'e kant sette kin, sis mar. Dat is it stomme derfan.
Oh ja. Dan woe ik even wat útlizze hoe't ús brein wurket. As wy fan A nei B, we wolle in bepaald gedrachspatroan derút ha, oft it no iedere jûn sjips is, of wit ik folle, dan wolle we soms fan dat frjemde gedrach, sa fan net mear sjips keapje, want as it der net is, ja dan kin ik moai rêstich troch it hûs rinnen gean, mar dan kin ik net sjips ite. As ik dat in tiidsje folhâld, in pear wiken, hè, salang't it net echt in swier ferslaavjende stof is, dan kinne we fan it gedrachspatroan a nei b. Sa lang as dy ferlieding, omdat jo gewoan binne om iedere jûn dat soart apparaten wer oan te setten en toch even wat ôf te hanneljen. En hjir komt noch by, in twadde ynsicht is, as je jûns oan it wurk gean, dan moatte je wer even skerp wêze, dus dan gean de hersenen wat ekstra adrenaline oanmeitsje, yn plak fan ûntspannende stofkes as serotonine, endorfine, hè, dy't je lekker ûntspannen meitsje, hè, sadat je ynsliepe. Dus der is eigentlik in dûbelde reden, it gedrachspatroan der wat út helje, en ek wer nei it sliepen ta wer wat ûntspannen rjochting de nacht gean. Gean. dat hat noait drekst effekt, hear. Dogge je hjoed A, dan kinne jo wol fjouwer wiken wachtsje tot B dêrop folget, dat dat wat effekt soe kinne hawwe. Mar goed, we binne in bytsje oan it ferkennen, hè, dus mei de sjef wat prate oer wat minder oeren. En no wit ik noch net oft it kin, want je ha foaral my útlein wat de ferlieding dan is, omdat je partner der is. Soe it kinne, op it wurk?
Uh, ja. Ik tink dat folledich ophâlde, dat dat net mooglik is. Want safolle fertrouwen ha ik net opboud sis mar by myn baan, dat ik gewoan fuortgean kin, dat ik dan wer weromkomme kin, sis mar. Mar. dus. mar myn funksje ha we wol op sich genôch minsken op. uh, en it soe fansels net ideaal wêze en ik tink dat ik bepaalde taken en projekten miskien wol út 'e hannen jaan moat, uh, omdat ik gewoan net sis mar belove kin wannear't ik dêr wer mei oan 'e slach gean kin. Mar as ik dat dan doch en my wat mear beperk tot de, ja, basiswurksumheden dy't binnen myn funksje falle, en minder alle ekstra dingen dy't ik dêrby naam ha, dan soe it wol kinne om miskien twa, miskien trije as se net hiel aardich binne. Per wike te wurkjen.
Oké. Dus it freget ynhâldlik wat keuzes. Hè, dan moatte je ek mei de leidinggevende fan wat lit ik falle, hè, sadat it net, wat faak bard is, dat minsken dan minder wurkjen gean. Mar dan moatte se noch alles yn dyselde oeren. dus dat moat wat feroarje. Hè, we ha wat mooglikheden yn 'e jûntiid, om net jûns tot flak foar it sliepen, hè, want dat is je eigentlik wat út 'e hân rûn, want yn it begjin wie dat net. Uh, ah, ja je hawwe it silen, yn it ferleden, je soene wer ris in kear ôfprate kinne mei freonen. Mar ik wit net oft jo dat drekst dogge, hè, want je binne no noch hiel kwetsber, dus it is wol in saak fan lytse stapkes nimme. Mar goed, om te zijner tiid ris wer ris in kear te silen. Uh, en it hurddraven, hoefaak diene je dat yn it ferline? En hoe holp jo dat?
Uh ja, ien kear per wike dus ûngefear en it holp my, ja, as yn ik wit net oft ik it echt murk sels, ik wit wol fansels dat fysike beweging gewoan goed is en endorfine stimulearret et cetera, et cetera. Dus ik wit dat it goed foar my is, ik ha net per se dat ik dan merk fan oh no giet it ynienen folle better ofsa. Uh, mar wat ik wol, ik moat earlik sein, dat as ik moarn gie, wat ik faak dan die, dan murk ik júst dat ik dêr dan eigentlik middeis wat slûch fan waard sis mar. Uh, dus dat ik dan tocht fan oh, fysyk wie ik dan wurch en dan murk ik dat ik middeis júst in bytsje slûch waard miskien ofsa. Ik. Ofsa. ik siet al te tinken, miskien moat ik it dan mar ris jûns dwaan ofsa, ja, sokssawat. dus ik. Ik wit net oft dat in hiel soad ferskil foar my makke per se. Mar om dan werom te kommen op sis mar, dat silen mei freonen ensa. Uh, ik ha faak wol dat ik mei bepaalden fan myn freonen júst eigentlik enerzjy krij fan it selskip fan hun. en it silen derby ek fansels, dat is ek gewoan hiel leuk. as yn, ja, je lichem wurdt wat mear útput miskien, mar mentaal laad ik dan faak júst wer in bytsje op. Uh, en dan kin ik dêr bêst wol wurch hinne gean en tinke fan oh ik ha hjir helemaal gjin sin yn, mar eigentlik úteinlik wit ik dat harren selskip my wer oplapt, sis mar. Dus dat is wol, tink ik, wol yts moais om te besykjen wer deryn te krijen.
Ja. Seker, it foarútsicht, it op it wetter wêzen, stiet ek wol bekend as ûntspannend. Tagelyk mei oerbelêstingsklachten moatte je dat hawwe, dus dêrom neam ik it ek, mar it giet ek om dyn fêst patroan, hè, de pauzes nimme, de lêste oeren foar it sliepen net mear adrenaline omheech bringe troch dingen. Oh ja, dat ferjit ik noch even, want ik ha noch net. Hoe is it mei jo kofjegebrûk? Om even in sydstrjitte te bewandeljen.
Dat is mear wurden, mar ik bin neffens my net ferslave oan kofje. Dus it is mear gewoan, ik dronk it altyd gewoan foar de lekker. En toen op in gegeven momint murk ik dat ik hiel slûch waard, doe gie ik it wol hieltyd mear drinken. Mar ik ha it idee dat kafeïne noait echt in hiel soad foar my docht, dus dat ik dan asnoch net ynienen in bom fan enerzjy krij. Dus ik ha noait, dat die ik dan wol wat mear omdat ik wit, oh ja ik sil der wol yts wekkerder fan wurde, mar in hiel grut ferskil makket it net, dus bin ik der net hiel bot misbrûk fan meitsjen gien.
Nee. Mar it is wol bekend dat in hiel frjemd mechanisme fan kafeïne, want it jaacht in bytsje op, hè, dat hoege we ek net te grut te meitsjen mei elkoar, mar dat by de klachten dy't jo ha, dat minsken wat mear kafeïne brûken gean en dan is faak wol de oerweging, bring it wer wat werom nei wat it wie. En wat wie it oarspronklik by jo?
Uh, ik tink, as yn op it wurk is it wol gewoan in kopke kofje of twa per dei. Omdat je dan yn dy pauzes gewoan, is it soart logysk ofsa om dan kofje te drinken. Dêrfoar ha ik noait per se kofje dronken, dronk ik it mear gewoan foar de lekker. No ja, sis mar. Cappuccino'tsje sis mar, omdat ik tink, oh ja, lekker, in cappuccino'tsje. Mar net per se fan oh, ik moat no kofje ha. Ik die dan twa kopkes.
Nee. Hè, dan sitst op twa, trije, fjouwer, dan is dat ek allegear prima. En yn 'e jûntiid, drinke je dan noch kofje?
Uh, as ik wit, no ja, as ik dat mysels fertel, ik moat hjir moarnier noch mei dwaande sis mar, en ik ha dan mei deadlines fansels wol wat mear te dwaan, dan nim ik jûns noch wolris in kopke kofje, ja.

Ja. Ja. Ja, dus dat is dan ek, hè, om de kofje jûns, it wurkjen jûns, hè, de byldskermen, net de lêste pear oeren de dei wat by je delglide, miskien nochris even om in oer as healwei njoggenen de wask fouwe want je ha trije bern. Miskien ha jim it goed regele en docht je man dêr ek in hiel stik yn.
Ja, je bliuwe dwaande.

Uh, ja, we wurkje dus beide wol sawat fulltime. En dêrtroch, dat wie yn it begjin, doe't ús bern noch wat jonger wiene, minder sa. Doe ha we beide wat minder dagen dien. Mar oer it algemien dogge we it reedlik gelyk op. Dus we ha no beide it wer opboud nei sawat fulltime en dêryn ha we dus wat mear dat wy weromfalle moatte op opfangmooglikheden. Uh, en kwa húshâldlike taken dogge wy dat ek wol reedlik gelyk op. No is it dus de ôfrûne moannen west dat ik dêr gewoan eigentlik minder enerzjy foar ha en dat, sûnder dat it per se besprutsen is, myn partner dêryn wol yts mear yn oppakt hat. Oppakt hat. uh, mar, bijvoorbeeld, foaral it itensieden doch ik no eigentlik net sa'n soad, omdat ik dan, as ik weromkom fan myn wurk, dat ik gewoan dêr echt op dat momint gjin enerzjy mear foar ha. en dan letter op 'e jûn, dan wol ik noch wolris wat skjinmakkluskes of inderdaad wat wask opteare, allegear dat soart dingen. Mar echt it itensieden is wol altyd in grutte taak dy't no foarnammentlik troch myn partner dien wurdt.
Joech dat itensieden wat enerzjy, of wie dat eigentlik altyd al in ding omdat je net sa'n itensieder binne? Dat je tochten fan, noh?
Ik fyn itensieden wol leuk, mar ik fyn it sa, dat je wer betinke moatte wat je itensiede, fyn ik dan sa muoilik. Dat elke dei wer wat nijs betinke moatte en dan moatte je wer boadskippen yn 'e hûs helje en dan moatte je wer miskien fan te foarren bestelle en. Dan moatte je in plan meitsje fan de hiele wike, en ik bin dêr noait sa fan. ik ha dat noait leuk fûn, nee. It itensieden sels, om dan echt even ergens yts leuks fan te meitsjen, koe ik wol fan genietsje, mar no fiel ik dat ek noch as in ekstra taak. En foaral dan dy earste stap fan oké, we moatte no nei de profyzjekast, sjen wat ha ik yn 'e hûs, en dan mar yts dêrfan meitsje. Dat fielde wol hiel muoilik oan, dan ha. En yn it wykein woe ik dat noch wolris dwaan, mar ek yn it wykein wie der dan fansels wer mear te dwaan mei de bern en oare kluskes om it hûs en dan ek, wie sa'n dei lang, en it itensieden dêrnei muoilik.
Ja. Dus as jo sjogge nei de taakferdieling, dan, want skynber kin jo man dat ek yn syn skema meinimme, soenen dêr noch dingen yn feroarje moatte? As jo wer wat yn balâns binne, hè, no is it natuerlik wat mear by him komme te lizzen.
No ja, stel, yn in situaasje dy't foar my net ideaal is, stel it is sa dat ik de kommende jierren, ûndanks dat ik op in gegeven momint wer hersteld bin, minder wurkje moat, minder dagen per wike wurkje moat. Uh, dan soe ik it wol wer earlik fine om dan op dy manier wer even wat taken ekstra oer te nimmen fan him. Omdat we it oer it algemien reedlik fifty-fifty dien ha, omdat wy ek fifty-fifty wurke ha, mar stel, hy moat mear wurkje, en dus ek mear fan de finansjele lêst komt by him, dan soe ik it earlik fine as ik dan mear fan de húshâldlike lêst nim. En. En no ja, as ik dan dus minder dagen per wike wurkje, liket my dat ik dan dêr ek wol wer de romte en de tiid foar hawwe moatte soe.
Uh, as je sa sjogge nei wat dogge je oan ûntspannende dingen, welke dingen binne der dan op dit momint wol? It hurddraven is der wat by bleaun, dat diene je ien kear yn 'e wike, it silen is al in tiidsje net gebeurd en dat gebeurde oars ynsidinteel, hè, in oantal kear yn it sylseizoen begriep ik. No bin ik even kwyt, wat wie it oare ek hast? Je seinen noch yts.
Uh, dat wie ek foaral kwa beweging, dat ik gewoan nei wurk ta fytste. Mar foar de rest.

Oh ja, tweintich minuten, oh ja, dan kinne je it wurk wer wat achter je litte.
Ja, kwa fierder inderdaad, wat ik dan noch wol doch kwa ûntspanning foar mysels, sjoch, oer it algemien ha ik júst wannear't ik thús bin wol it gefoel fan ik moat no noch mear myn bêst dwaan foar dit en dit. Mar as ik merk dat ik hiel emosjoneel wurd, lilk of fertrietlik of wat dan ek, en it slagget gewoan allegear net mear om op in normale manier deselde prikkels te ferwurkjen, dan besykje ik even in kuierke te meitsjen. Omdat ik ek wit, yn dizze steat bin ik allinnich mar in lêst foar it húshâlden fan myn bern, foar myn partner. Dan is it net earlik om dat mar troch te setten en troch te lûken. Dus dan besykje ik om even in bytsje wer ta mysels te kommen, besykje ik even in lyts kuierke te meitsjen.
En ha je it idee dat dat jo helpt?
Uh, ja. No bliuwe fansels, mei sa'n kuierke gean de ferfelende gedachten allegear net fuort, mar dan binne der wol even wat minder prikkels en is myn holle wol even yts minder dwaande mei oké, en ik moat dit en ik moat dit en ik moat dit en ik moat dit. Dus op dy manier, ja, ik merk wol dat ik dus wat mear ta mysels ta kom as ik oan it kuierjen bin.
En de ferfelende gedachten, dan ha we it wer oer de prikkelberheid, fan wêrom ik altyd? Of?
Ja, dat, en ek wol skuldgefoel, foaral dus tsjinoer myn gesin, fan ik kin dit net mear dwaan en se moatte op hun teannen om my hinne rinne en gewoan, no ja, de lêst dy't ik dan foar myn gefoel op myn gesin útoefenje sis mar.
Ja. En welke dingen binne der wêrfan't jo sizze, dy jouwe my no neist it silen en dy oare dingen dy't je beskreaune, goh, as ik dêroan werom tink, dat jout my enoarm folle enerzjy? Wat fyn ik leuk?
No ja, doe't it allegear noch slagge op it wurk sis mar, fûn ik it wol leuk om, uh, gear te wurkjen mei minsken yn leuke projekten en dêr dan wat moais yn del te setten. En uh, ja, op dy manier, as dat slagget en je sette ergens in soad wurk yn mei elkoar en dan helje je hear dan ek wol wer de foldwaning út sis mar.
Ja. Hè, dus as jo wat minder wurkjen gean, dan is it wol goed yn 'e achterholle dat je net in pakket fan taken krije wêr net
Nee, wêr net in soad, ja, beleaningsgefoel út weikomt. Ja, dat, en inderdaad dus wol ek it ôfsprekken mei freonen, gewoan, net iens per se yn in sylsetting, mar gewoan uh, tiid bestede mei freonen en dan goede gesprekken hawwe en dan, ja, dat joech my wol echt enerzjy.
Ja. Je hiene it al wat opsocht, we ha even dat bytsje ferkend no fan goh, wat soene der wat dingen dwaan wêze kinne, hè, mei de bern ha we even lizze litten, want dat is foaral it fiergesicht no. Mar uh, jo hiene wat opsocht fan goh, dat past wol wat yn in burn-out. Watfoar ferwachting ha jo, ferwachtings ha jo, hoe lang dat dit duorjen giet?
Uh, no ja, ik ha wol it idee dat ik dus no folledich foar de, hoe noem je het, no, helingsproses sis mar gean wol. En omdat ik dêr wol, no ja, op sich ree bin om dêr aardich wat opofferingen yn te dwaan, hoopje ik dat ik wat mear oan de lege kant fan it spektrum sit, mar dan sit dy noch altyd wol op in oantal moannen dat je gewoan net sa'n soad dwaan kinne tink ik. En fansels ik tink ek wol echt in perioade fan wat, miskien meardere jierren, wêryn't je it allegear wer stadich opbouwe. Ik tink net dat ik oer in jier alwer op itselde nivo wurkje kin as dat ik foar myn burn-out siet.
Oh, dat is hiel moai. Bysûnder, want hiel folle minsken moat ik útlizze fan goh, dy ha dan de ferwachtings no, dan doch ik dy klus en dy klus en dan twa moannen letter opfleane, wêrom is it no noch net better mei my?
Ja, mar sjoch, it leafst soe ik dat allegear op dy manier sjen wolle, mar ik ha wol safolle foarûndersyk dien, ik ha ek op sich wol freonen hân mei fergelykbere situaasjes, wêryn't je dan op in gegeven momint dan, no ik tink dat ik dan no wol in soart fan berêsting ha dat te gau dit proses troch wolle allinnich mar negative gefolgen hawwe kin op it resultaat. Dus ik tink dat ik dêryn noch wol, no ja, soart fan op foarbereid bin. Leuk fyn ik it net, mar ik, ja, de sifers leagenje der net om sis mar.
Nee, en de falkûlen, dy lykje jo wol wat yn byld te hawwen, al kinne dy ûnbewust je toch noch, kin dat toch noch parten spylje, is dat der net drekst in beleaning komt, fan ja mar no ha ik al fjouwer wiken jûns de kompjûter net oan hân en wêrom herstelt dat net.

Júst dy tinkwize is faak ien fan jo fijannen, want dat is ek wer in bepaalde druk dy't je dan wer organisearje.
Mar, as yn, dus, sis mar, as ik dus in moanne lang niks doch, dan fiel ik wierskynlik noch hieltyd deselde fermoeidheid en prikkelberheid sizze jo dan dus, tink ik?
No, it ferfelende is, by dit soart klachten, lit it sich, it ferrin fan, hè, dat jo op in gegeven momint sizze fan god, it wurdt wat minder of ik ha fan 'e wike al twa jûnen hân, hè, opiens samar yn sliep foel, is mear in foarspeller dan dat je op foarhân sizze kinne dit duorret trije moanne en dan komt dy faze en dan komt dy faze, dat is faak in hiel persoanlik ferhaal, en lit sich foarôf hiel lêstich foarspelle. Sommige minsken blykt it toch, achterôf, binne de klachten hiel grut, mar dat it toch in lytse oerbelêsting is mei even mei wat dingen te dwaan, dat je merke dat toch wer wat better giet, en by oaren binne je soms ferbaasd dat der nei trijekwart jier noch mar minimale ferbettering is. Hè, ik jou wolris, ik fergelykje wolris mei in oaljetanker, dy goait it stjoer om, dan liket it in oaljetanker te wêzen dy mar hiel langsum en stadich in oare rjochting út giet.
Mar, uh, want jo sizze oké, jo kinne in oantal dingen dwaan, en we ha no besprutsen, ik kin myn laptop gewoan op 'e keamer lizze as it jûns wurdt en we ha wierskynlik de situaasje dat ik wat minder wurkjen gean, mar wat kin ik dan noch mear sis mar echt as praktyske dingen dwaan om te soargjen dat ik, no ja, om safolle mooglik dat proses te helpen?
No, praktysk, wat ik yn syn algemienheid, want de rest is ferkenning en hoe binne jo bern, en dêr ha we noch net op trochfrege, en spylje der klachten by de bern, of ha se ADHD of wie der wat oars oan 'e hân. Uh, mar yn it begjin is it eigentlik in oantal foarse stappen werom, hè, in overweging fan kin ik mei wat minder wurk it rêde. Of ha ik wat mear nedich en moat ik earst eventsjes in koart tiidsje yn de syktewet, om fan dêr út in oare rjochting oan te jaan. Hè, dat binne allegear wat. No bin ik even kwyt, wat wie jo fraach no presys oan my?
No, wat ik as praktyske dingen dwaan kin?

Dus as jo, wat jo dogge bijvoorbeeld is hiel goed, hè, je binne koartôf nei de bern en je nimme dêryn even, je oerlizze mei je partner want je kinne net samar fuortrinne, en je gean in kuier, wêrtroch je even de kâns nimme om wat ôfstân te nimmen en tinke fan, en tsjin jesels sizze fan, oh, dêr moat ik even wat om tinke, en in kuierke bringt ek even wat ûntspanningshersenstofke, hè, de adrenaline giet wer wat omleech. Dat is prima. Mar dy kuier brûke foar wat bist stom beuzich, wat bist stom beuzich, wat bist stom beuzich, is net helpend.

Hè, dus dan ha we twa ferskillende foarmen fan kuierjen. Dus it is, yn begjin, mei dit soart klachten is it altyd akseptearje, akseptearje. It is wat it is, en foarlopich is dit it. En dat ek útlizze nei de partner.

Dus ek net tefolle mysels, uh, no ja, ferwite miskien.
Nee, nee. Want dat krûpt der stikem toch wol tusken uh, mar it is net handich. Wat bystjoere wol. Wat helpt, hè, en dat sit faak yn de hiele lytse eenvoudige dinkjes.

As even ôfstân nimme troch in kuierke te nimmen, of even uh, sizze fan god, ik gean even de badkeamer troch. Hè, dat kin ek, hè, dan ja, der is in húshâlding mei trije bern dus dy ûntspanning moat soms ek yn praktysk rendemint fûn wurde. Dus it optearen fan handoeken, hè, dat jo man even wit dat hy even, even de drokte fan de bern. Hè, dat kin ek, hè, dan ja, der is in húshâlding mei trije bern dus dy ûntspanning moat soms ek yn praktysk rendemint fûn wurde, dus it optearen fan handoeken, hè, dat jo man even wit dat hy even, even de drokte fan de bern, hè. Yn in gesinssituaasje sit ek, mar dat herkenne je sels wol wat, as de bern thúskomme, dan moatte se sich wat úttjirgje of wit ik folle, en dat kin soms yn prikkelberheid, dus as jo dan even wat ôfstân nimme kinne, prima. En ôfstân is soms hiel betreklik, dat kin inderdaad even de tún yn en it ûnkrûd tusken tsien tegels weilûke en dan wer binnenkomme. Net. Net streng foar je wêze en in akseptearjende hâlding is, dat ik werhelje ik hiel faak. Dit is it foarlopich, hè. in. In stressysteem dat út balâns is, dat is net drekst wer yn balâns. Balâns. hè, fan wêrom is it no noch net goed. No doch ik dit allegear al.
Oké. En uh, no ja, dit wie dan in bytsje in oriïntearjend gesprek fansels. Kinne jo my wat fertelle oer wat dan no de ferfolchstappen binne?
Ja. Sjoch, de húsarts dy hat no earst trochstjoerd om inderdaad wat te oriïntearjen. No, wat ik, ik ha in oantal befinings út dit gesprek, hè, wêr't we even fierder nei sjoen hawwe, want dat kin in húsarts noait yn in konsult fan tsien minuten dwaan, is uh, spilet hjirûnder ek in depresje mei. no. No, dat kinne we eigentlik wol fuortstrepe, want dat hat oare symptoamen, hè, je sjogge der net te meager út. Ik ha net goed trochfrege op de ytlust, hè, by in burn-out sjogge je wol, dêr wurde je net blij fan dat dat sa is, dus dêr meie bêst wol wat tryste gedachten by sitte, mar dat slacht net troch. En it patroan ek, sa't jo jo levenspatroan beskriuwe, kenmerkt sich dat net foar in depressive stoarnis. Dus dat kinne we fuortstrepe. Dus dat ha ik in bytsje dien.
No, dat is in opluchting.
Ja, wiene je dêr toch wat bang foar?
Ja, as yn, foardat ik in burn-out hie, hie ik noait sa bot lêst fan hiele negative gedachten. As yn, ja ik wie wol dwaande mei dat perfeksjonisme, mar dat slagge oer it algemien dus ek wol. Uh, en no, dit wie wol de earste kear dat ik yn dy oanrekking kaam mei dit soart, ja, swiermoedichheid wol en ja, dan binne je toch wol bang dat it fierder sit, djipper sit as dat je earst tinke, sis mar.
Dus as je wat langer mei ien prate, dan sjogge je de gemoedstoestand wat bewegen, hè, wat se mei in muoilik wurd affektmobiliteit neame. No dat is by jo, ja, dat meie je wer ferjitte, mar klinkt wol hiel deskundich, mar dat beweecht wol. ik ha in oantal dingen wat trochfrege, hè, binne der deawensgedachten, mar ek it sliepen. hè, by depresjes sjogge je foaral it ier en betiid klear wekker wêzen mei sombere gedachten. En wat je mear by oerbelêsting of burn-outachtige diagnoazes sjogge, is dat dat ynsliepen en dat wekker wurden, dan sjit dêr dan de line wer omheech. Hè, mar jo beskriuwe eigentlik mei jo sliepen, dat jo moarns dan hast der net út te brânen binne, want dan komme je wurch út bêd. It is wol sa, dat dit soart oerbelêstingsklachten, kinne soms hopeleasheidsgefoelens jaan. Hè, dêr kin úteinlik wol in depresje út groeie, hè, mar dêrfoar binne je, liket it op dit momint.

Dat kin natuerlik, psychysk helpferliene is, uh, in earm is brutsen of de earm is net brutsen, hè, myn fakgebiet is yn dy sin, dat kin op in gegeven ogenblik, kin dat toch wat voortschrijdend inzicht wêze dat der wol wat dingen ûnder sitte. Dat oare wêr't ik nei sjoen ha, is goh, moatte we wat sjen nei trochferwizing, dat. Dat breidzje we net rûn yn dit iene gesprek, hè. dêrmei dogge we ek net, want je moatte toch sjen nei dy praktyske leefmaatregelen. It feit dat jo fiif jier lyn, yn 'e studintetiid, ek al wat oerbelêste. En no ek, soe kinne wêze dat der echt hiele strukturele tinkfouten yn 'e holle sitte, dy't iedere kear wer dit soart dingen feroarsaakje. Dat soe kinne. mar ik soe earst toch in oantal begeliedingsgesprekken dwaan, hè, ek op dy praktyske saken dy't toch nedich binne. En mocht dan toch dat oare wat dúdlik wêze, dy tinkfouten, dan soene we fierder sjen moatte fan is in psychologyske gedrachsterapeutyske behanneling, hè, en dat is in muoilik wurd foar in bepaald gedrachspatroan, mei in psycholooch útfûgelje wat iedere kear wer liedt tot dy klachten en dat helder krije en dêr dan oare dingen. Hè, dan gean je wat mear op de psychyske kant. Hè, en we sitte no oan de, wat jo ek sizze, kinne jo praktyske tips jaan en wat ynsicht fan wat kin ik ferwachtsje fan dit soart klachten, op dy tour sitte we no.

Dat soe eigentlik in ferfolchstap kinne wêze. dat ha ik dan net hielendal dúdlik omdat in oantal dingen, hè, in jonge mem, ambysjes op it wurk, beide folle wurkje, uh, dat binne eigentlik objektyf, hè, faktoaren dy't we allegear wol snappe dat soms wol wat oerbelêsting op 'e loer lizze kin. En seker as dan yn 'e persoanlikheid, sa't wy dat wat útfûgele ha, yts sit fan no, ik moat toch wol altyd wat lek, dan binne dêr foarbylden fan, dan. Dan hoecht noch net altyd in gedrachsterapybehanneling, want soms kin it mei wat ynsicht en eigentlik wat dingen wat bystjoere en dan hat de tiid it nedich om wer wat yn evenwicht, kin dat ek wol foldwaande wêze.

No, dat soe my op dit momint wol in idee lykje as jo, want dat is yn ús fakgebiet ek altyd, je moatte in bytsje in klik mei my ha.

Want oars dan sykje we in oar foar je.
Ja, ik fyn it oant no ta in fijn gesprek en ik soe dan graach net te folle minsken dêryn hawwe wolle.
Nee, dat sizze de measte minsken. Mar goed, soms dan sizze se bijvoorbeeld, ja, jo binne wat in âldere man en ik bin in jonge frou, binne der ek froulike helpferlieners of soms binne de klachten ek wol wat mear fan oare aard, dat it nofliker kin wêze, mar as jo sizze it klikt sa, dan moatte we foaral net feroarje.
Ja. En, want watfoar tiidskema sit ik dan in bytsje nei te sjen? Wannear soene we dan mear dúdlikheid hawwe en uh, moat ik no drekst al it gesprek oangean mei myn wurknimmer? Of moatte we earst noch mear dingen yn 'e kaart bringe? En, no ja.
Ik soe in oantal, oantal stappen wol no drekst dwaan, want, sjoch, no sa trochgean, jo komme, omdat jo tinke it giet net goed mei my. En by, oer it algemien wit ik, as psychysk helpferliener, ien komt, dan ha je al in tiid ompankoeke, no dat moat oars en wêrom dit, en der binne al wat dingen probearre, mar op ien of oare manier slagget it net. Dus dan tinke je fan no, ik rêd it sels net op, ik ha in klankboerd nedich, of.
Ja. Dus no al wol begjinne mei gesprekken mei myn wurknimmer, wurkjouwer bedoel ik, en dan uh, no ja, ek wierskynlik al wol it gesprek begjinne mei myn partner, uh, en dan hooplik witte we oer in pear gesprekken noch wat mear oer it byld fan de, uh.
Ja. En dan noch even, want ja, je binne kwetsber, lukt dat allegear? Om dat gesprek oan te gean mei de wurkjouwer? Of sizze je even, ik moat wat gas werom, ik moat wat minder wurkje, of ik moat even in fjirtjin dagen derút?
No ja, it is al wol, as yn, ik ha al wolris in gesprek hân mei myn wurkjouwer oer hoe't it no giet, want no ja, it gie dus al langer net goed en dat murken sy op it wurk ek wol, dus dat. ik ha wol in gesprek hân en ik ha doe ek al wol meidield dat ik it idee ha dat ik wat tsjin in burn-out oan sit, dus ik tink dat se it wol wat oankommen sjogge. Uh, en no ja, ik tink dat it gesprek wol goed komt. Uh, it is foaral, ik bin benijd nei de útkomst derfan. Ik sil seker besykje om, no ja, in útkomst te krijen mei sa min mooglik oeren, mar no ja, it moat fansels ek noch wol hâldber wêze foar hun om my yn tsjinst te hâlden.
In oerweging, mar jo binne no op dit trajekt, is om even in pauze deryn en tydlik wat, hè, om ek even te sjen, want foar itselde merke je troch tydlik even wat druk derôf te heljen, dat dat sich wol wat, dat soe hiel prachtich wêze, al in bytsje hersteld, jout wat oare ynsichten. Hè, dus dan net drekst hiele grutte besluten te nimmen.
Dus wat fakânsjedagen opnimme ofsa.
Nee, dêr rêde we it net mei, dat soe ik je graach ûntnimme, mar om tydlik even, mar ja, jo wurkje yn 'e finansjele wereld en dêr ha ik gjin ferstân fan.
Ik ha sels ek noch net helemaal sjoen nei wat hjir oeral skreaun is sis mar, yn ús regleminten ofsa. Ik moat der noch wat mear nei sjen tink ik.
Ja. Hè, mar je kinne ek even ôfprate dat je tydlik it oantal wurk, dat wat miskien oeren wurkjen gean, of in projekt falle litte, of, hè. Hè, of dat je wat mear rûnrinne op je wurk terwijl je minder belêste wurde, al is dat faak ek wol in yngewikkeld ding omdat kollega's gewoan wend binne om je te freegjen, dus dan.
Sille we gewoan wat opsjes útsykje, ek even basearre inderdaad op wat der mooglik is, wat der al dien is. En neffens my ha ik ek ien kollega dy't, ik mien dat dy ek inderdaad in tiidsje derút west is mei in burn-out. En ik sil dy dan miskien ek ris freegje hoe't dy it dan oanpakt hat en dan kin ik dat even meinimme nei it gesprek en dan gewoan sjen wat der fanút hun mooglik is en wat net.
Ja. En je neame je man noch, wat soene je mei him besprekke wolle?
Ja, ik tink foaral dat akseptaasjegedeelte, fan no ja, de kommende tiid is dit gewoan hoe't it is. Is en dan, no ja, dit is hoe't ik deroan wurkjen gean en dit is wat ik no wit en hooplik witte we ynkoarten mear. En dit is hoe't ik no stappen setten gean om te foarkommen dat ik jim tefolle belêst dêrmei en. En dus dy, no ja, wat se seinen, oer ôfstân nimme, even wat oare dingen dwaan. En dat ik dan hoopje dat it úteinlik, no ja, wer wat mear weromkomt en dat ik dan ek wer, no ja, miskien dat ik dan earst, no ja, dat is fansels allegear hypoteze, allegear spekulaasje, mar yn elk gefal.
Line oan him útlizze dat it foarlopich sa bliuwt, de taakferdieling foar safier dat dat foar him wat op te bringen is, hè, in oantal taken wat mear by him te lizzen, sadat je wat mear kâns ha om eventsjes ôfstân te nimmen troch in kuierke en dat soart dingen. uh. Uh, nei de bern ta soe ik net te folle sizze, mem is mominteel dit of dat, want bern dy ha net de neiging om dan hiel erch te foegen, mar dat, yn in oare balâns, bern binne gewoan bern. Dus dêr net te folle, hè, dan bist better ôf troch even te sizzen, uh, moatst mar even dêr sjen, mar mem moat no eventsjes de badkeamer dwaan of mem moat even, hè, dus datst it wat mear yn dy dingen ynboust. Dy oare dingen, dêr soe ik wol in bytsje foarsichtich mei wêze om drekst grutte syltochten, allegear syltochten, of wit ik folle, want op dit momint binne je sa kwetsber as in doar, sa'tst it beskriuwst. Miskien sis ik it wat te plat, hear, mar.

No, ast beskriuwst datst wat gûlerich bist en uh.
Dat is ek net leuk om dan dêrnei te sjen.
Nee, nee, en dan wolle je te folle. Hè, dus ast foarlopich, uh, wat kuierest, wat ôfstân nimme, uh, de wurkdruk ferminderje op it wurk, no dan bist tot ús folgjende ôfspraak bist al in hiel ein hinne.

En uh, de jûntiid noch eventsjes. Ja, as it kin, uh, dy ferrekte laptop net mear iepen. En seker net de lêste twa oeren foar it sliepen, want it is echt in resept foar de adrenaline omheech bringe en yn sliep falle. En we witte allegear, ast ienkear yn 'e ienslieperij, dan giet it yn in loep en dan giet it hiel lang troch. Want dan bliuwe dy hersenen mar steeds wer derút fleanen. En ast dat wat trochbrekke kinst, dan nimt it herstelfermogen ek wer wat ta.
Dat bin ik wol fan plan inderdaad.
No, dan ha wy hiel wat besprutsen foar sa'n earste gesprek.

Ik woe jo graach oer twa wike wer sjen, as dat wat skikt. Dan pak ik de aginda der even by. En dan planne we dat even yn.
Helemaal prima.
Noch in lêste fraach, of is it sa klear?
Nee, ik ha wol in dúdlik byld oer hoe't it no fierder giet.
Moai, no, graach dien.
Dankjewol.